No, goeiemiddei.
Goeiemiddei.
Wat skeelt deroan?
No, in hiel soad. Sinds fan 'e moarn, sûnt fan 'e moarn, ha ik hiel erch lêst fan myn búk, rjochts ûnderyn eins. Uh, in hiel soad hevige pine. It is ek wol te fielen by de nâle eins. Eins, mar ja, ik fiel my net lekker. Lekker. ik fiel my mislik, ik ha hjoed al twa kear oerjûn. Ik ha probearre te iten, mar dat slagge net echt. Echt. ik ha dat metien wer útspuid en ja, sinds it brochje ha ik ek gjin iten mear hân. it slagge my gewoan echt net, want de pine is gewoan echt te heftich en ja, it wurdt ek hieltyd slimmer, ek by it beweegjen en by it hoastjen en wannear't ik djip sykhelje. En eins ha ik echt wol it gefoel dat ik elk momint wol flaufalle kin.

Ja, dus do fielst dy hiel siik, hè?

En wannear is dy pinebúk no begûn?
Ja, eins sûnt fan 'e moarn.

Fan 'e moarn krige ik der lêst fan, ja.
Waardst dermei wekker, of?

Want, en juster wie der noch neat oan 'e hân? Toen fieldest dy noch helemaal yn oarder?

Ja.
No, ik sjoch ek wol datst in protte pine hast. Hè, en ik wit net, hiest ek noch de temperatuer opmetten fan 'e moarn?
Ja, ik ha noch efkes temperatuer metten en ik kaam út op achtentritich punt ien, dus.

Ja, plasse giet noch wol. Ik tink dat dat wol prima is, mar ik ha foaral hiel erch lêst fan 'e diarree. Ik ha ek al.
Safolle diarree?

Oh ja. Hè, want wiene der ek noch oare minsken yn dyn omjouwing siik? Of bisto eins de iennige?
Ja, no, der binne altyd yn ús omjouwing natuerlik wol minsken siik.

Nee, dit is eigentlik, do bist eigentlik de iennige dy't safolle pinebúk hat.

Nee, dy gean wol reedlik op sich.
Dat giet wol reedlik?

Uh, nee. Neffens my net, nee.
Nee. En it plassen is net pynlik, hoechst net faker te plassen op de moarns?

Oké. En uh, de pine, hè, do seist, it sit by de nâle en foaral rjochts ûnderyn de búk. En strielt it fierder noch út nei de rêch, of?
Uh, nee. Ik tink, ja, ik ha it foaral dus rjochts ûnderyn 'e búk en by de nâle, mar dat is, dêr fiel ik it it meast.

Ja, ik bin brocht.
Bist brocht.

Ik, it die te folle sear.

Ja, dat die wol sear, ja.

Dan sietst tsjin it plafond?
Ja, dat die echt, dat wie net fijn, nee.

Nee.
Oké. En bist yn it ferline alris operearre yn 'e búk, of hast dyn bline darm noch?

En yn it ferline hè, hast toen dit ek wolris hân of is dit helemaal nij foar dy?
Dit is bêst wol nij foar my.

Ja, dat snap ik.
Want it docht sa sear en dan wol ik wol de júste medikaasje nimme kinne ensa.

No, witst, it is in bytsje de fraach, hè, oft it wol mei medikaasje kin.

Ja. Dat is even skrikke tink ik.

Hè, want watfoar sifer soesto oan de pine jaan? As nul gjin pine is en tsien it alderslimste watst erfare kinst?

Ja. Hè, dus yn elts gefal moatte we sjen, hè, as it net in blindedarmontsteking is, hè, want as we dêroan tinke, uh, dan uh, hè, dan moat der noch even in oare dokter yn it sikehûs nei sjen.

Hè, dus ik sil dy sa even ûndersykje.

En oanfoljend sille we dan ek noch even in fingerprikje dwaan, om te sjen hoe heech oft de ontstekingswaarde is.

Uh, en dan rop ik dy even wer en dan sille we even beprate, hè, as it nedich is oftst even nei it sikehûs giest. Of dat we it wol oansjen kinne.

Ja? Dus wat my oanbelanget, hè, do meist wol even meirinne nei de ûndersykskeamer en dan even de búk even bleat meitsje.

En dan pak ik even myn stetoskoop en dan sil ik even fiele.
Is goed.

Ja, dogge we dat.

Ja, dat slagget.

Docht wol sear, mar it slagget wol, ja.

Oké. Uh, do leist op de ûndersyksbank, ik lústerje earst even mei myn stetoskoop. No, dan hear ik in normale peristaltyk. Uh, en vervolgens uh, perkutearje ik de búk, dus ik klopje even op de búk. En op it plak, hè, wêr'tsto dan ek al oanwiist hast, rjochts ûnderyn 'e búk, dêr is it pynlik. Dus by it klopjen hast pynlik, pine. En dan fiel ik foarsichtich even yn 'e búk, earst op 'e plakken wêr'tst gjin pine hast. Dêr hast dan ek, joust gjin pine oan. Mar op 'e, rjochts ûnderyn 'e búk, dêr joust pine oan en as ik loslit, dan joust ek pine oan.

En vervolgens freegje ik oan dy, lis ik de hân op dyn rjochterskonk, en dan freegje ik dy, kinst dyn skonk ek even optille? Dan dogge we even in wedstriidsje. Ik triuw him wer werom en do tilst him op.
Is goed.
En dan freegje ik dy, docht it ek sear yn 'e búk? En dan joust op itselde plak, joust de pine oan. Uh, no, en dat ûndersyk, hè, fan de ontstekingswaarde is ek ferhege, it CRP. Dus ik rop dy wer even wer werom en dan sis ik fan ja, it spyt my, hè, mar ik tink wol echt dat der in grutte kâns is datsto in blindedarmontsteking hast.

Hè, yn 'e, ja, medyske taal hjit it in appendisitis, mar dat meist fuortendaliks wer ferjitte.

En ik gean no even skilje mei de spoedeisende help, hè, mei de sjirurgy, om te freegjen oft se dêr ek eventsjes uh, de búk fierder ûndersykje kinne. Hè, dan meitsje se even in echo en se sille opnij even noch wat bloed prikke en dan wurdt der in beslút nommen, hè, oftst dan operearre wurde moatst of net.

En fanôf no is it belangryk datst even niks mear ytst of drinkst. Dêr silst ek helemaal gjin sin oan ha.

Ik kin it toch net binnenhâlde, dus.

Ja, hoopje ik ek.
Ja?

No, in protte sterkte.
Dankewol, dankewol.